Gean jim gong.

Ja, goeiemiddei, ik belje eigentlik omdat ik lêst ha fan uh, myn earmtakke en dan foaral de bûtenkant. As ik myn earm optil, dan krij ik echt in hiel soad pine en dat giet ek, no, benammen nei boppe ta, strielt it helemaal út. En no ja, eigentlik wol sa dat ik nachts der net op lizze kin en no, ik tocht toch mar ris even hearre wat ik deroan dwaan kin of wat it is, of uh.
Ja. Wurdst echt wekker fan 'e pine sis mar, ast dy beweechst?
Ja, sa slim is it wol, ja.
Ja. En dat spilet al in pear wykjes?
Ja, ik tink sûnt in pear wiken, inderdaad, ha ik der wol, ja, ja.
Ja, en it begjint echt by de earmtakke? Of?

Rjochting de skouder helemaal?

En dochst ek in bepaalde sport? Bist oan it tennisjen west, of uh?
Ik haw altyd, ja, ik haw ja, foarhinne wol tennist inderdaad.
Ja, mar de lêste tiid net mear?
Nee, de lêste tiid net mear, nee.
Nee, of hast in kantoarbaan en bist in protte beuzich mei de mûs? Hè, in protte bewege?
Ja, ik sit wol op kantoar, ja. Ja, it is wol myn rjochter, hè, it is wol myn rjochterhân inderdaad en dat is, no ja, wol myn
Ja, dyn mûsearm, ja. Ja.
Ja, ja.

Nee, dat fierder net.

Nee. Ik kin der fierder niks uh.
En kinst der wol oankomme, mar ast derop drukst, dan is dat ek ferfelend?
Ja, ja, presys, ja.

Nee, en nimst der no wat foar yn? Slikst parasetamol of?

Nee, dat helpt, helpt net foldoende sis mar.

Ja, sa no en dan ris.
Ja, ja, dan helpt it ek net safolle, want parasetamol moatst wol fjouwer kear deis twa slikke. En dat meist bêst in skoftsje trochbrûke. Want as ik dit sa hear, hè, soe it ek bêst yts wêze kinne fan in tennisearm, mûsearm, sayts. Hè, dus dat sjogge we wol faak. Uh, hast alris by de fysioterapeut west? Want dy kin faak ek in hiele protte dwaan foar in tennisearm.
Uh, no, ik rin wol by de fysioterapeut, uh, mar gewoan om uh, hè, ik ha ek wolris wat lêst fan de knibbels.
Ja, oké. Ha we it hjir noch net oer hân.

Nee, nee, hè, want sy kinne dat faak ek wol mei bepaalde oefeningen en beweging en, no ja, hoe noem je dat, masearje.
Ja, sa. Ja. Ja, oké.

in tennisearm, wat hâldt dat presys yn sis mar?

En al helemaal ast der dan wekker fan leist, dat is gewoan ferfelend. En uh, ik tink eigentlik dat it it bêste is datst even langskomst, datst yn ieder gefal in ôfspraak krijst. Want miskien is it ferstannich datst even wat ûntstekkingsremmers slikken giest.
Want it is in ûntstekking ek?

Oh sa, júst.

Hè, datst dêr even in pear kear deis fan slikke meist. En dêrneist dan de fysio raadplege.

No, nee, oan 'e bûtenkant net. Mar hè, de húsarts hat dêr wol wer spesjale trúkjes foar om te witten en te fielen wêr't it presys sit. Hè, faak kinst dan presys wol, wol fiele wêr't dat sa gefoelich is.

Hè, en mei sporten moatst der even in bytsje om tinke, datst der no net noch wer mear belêst.

Oh, dan wurdt it allinnich mar slimmer, as ik it no.

Oké. Oké, dat is wol even goed om te witten.

Ja, nee, ik soe de pine wol graach wat ferminderje wolle, dus uh, as dat, dan mar even net sporte.
Nee, hè, dus ja, kinst wol sporte, mar net te bot dyn earm belêste. Hè, no, tennis diest al net mear seidest, mar ast no fitnesst, tink ik dan even om dy oefeningen, hè, wat betreft, datst net te folle beweging hast mei de earm.
Ja. Ja, en dan mei it sliepen, ja.
Ja, foar no kinst even wat parasetamol nimme. Hè, dat mei gerêst, mar nim it dan wol even, hè, fjouwer kear deis twa yn. Dat helpt sowieso. En ja, kom even langs, dan kin húsarts even fierder sjen, dan kinst in kuerke krije. Hè, foar de diclofenac, dat is dan ek in kuer dy'tst dan krijst foar in wike ofsa sis mar. En de fysioterapeut derby, no, meastal knapt it dan snel wer op hear.

Nee, oké, dat is dan moai.
Hè, en as it hiel waarm is, dan ist faak ek noch wol fijn datst him even kuollest.

Hè, dan meist der bêst even in, ja, ik wit net oftst dat hast, in coldpack of even wat.
Ja, dat ha ik wol, ja.
Hè, even net rjochtstreeks op 'e hûd, mar doch der wol even in doekje tusken. Want oars dan krijst straks wer oare problemen.
Ja, sa. Nee, oké. Bêst. En ik haw ek, ik bin ek diabetespasjint, mar kin it dêr ek mei te meitsjen ha? Of stiet dat der los fan?
Nee, dat stiet der los fan. Ja, ja. Dat is tafallich pech ha, datst dit der noch by krijst.

Hè, mar it hat niks mei dyn sûker út te stean. Nee hear, nee.
Nee, gelokkich. Ik tocht, mar even hearre oft it sa is. Oké, nee, as ik dan even lânskomme kin, dan soe dat moai wêze.

No, lukt it dy moandei te middei?
Ja, dat slagget wol. Ja. Bêst. En dan, hoe let ha jim in plakje?

Ja.

Ja, no, hartstikke moai.
Tot dan. Goedzo.

Oant sjen, doeg.